No, goeiemoarn. Ik bin Johanna, ik bin de ferpleechkundige hjir yn it fersoargingstehûs en ik hie begrepen dat jo even in petear mei my ha woenen.
Ja, ja. Myn namme is Piter en ik, ja, ik hie inderdaad, dat wie ek sa, ja. Ik hie in petear oanfrege. Ja, ik woe even in gesprek hawwe want ik, ja, ik sit der toch net sa lekker mei. ik bin no in skoftke ferhuze. En ja, ast tachtich bist dan wurdst ek wat âlder natuerlik, ja. it is ek sa'n leeftiid natuerlik, ik bin wol faak ferjitachtich en der, ja, op in gegeven momint wie der yts, en dat hie dermei te krijen en toen tocht ik fan ja, dit is bêst wol lêstich. Lêstich. ja, dat hie in namme, no, ik wit it net mear presys, mar yn ieder gefal, toen tocht ik fan ja, dan bin ik echt ferjitachtich. En dan tocht ik fan no, ja, toen hie ik it der wol swier mei. Ik merk dat it no net sa lekker giet en ja, ik bin faak allinnich op myn keamer. Ja, it wol net sa lekker.
Nee. Want wêr komme jo oarspronklik wei? Wêr ha jo earst wenne?
No ja, ik ha wol wenne yn, ik bin opgroei as bern wol, yn Laaksum is dat. Dat is in hiel moai plakje dêr, wol te swimmen, ja.
Ja.
Ja, dat is wol in moai plakje dêr.
Mar dêr ha jo, dêr ha jo altyd wenne totdat jo hjir nei ta ferhuzen?
Uh, no, wol in skoft yn ieder gefal, ja, myn hiele bernetiid, mar dêrnei, ja, doe bin ik wol even ferhuze noch nei uh, no ja, nei Ljouwert. Toen ha ik dêr op 'e HBS studearre en dat wie wol even in ja, dat wie even in gedoch toen, ja. Ja, ik moast even ferhúzje natuerlik, ja, Ljouwert ha ik in skoft wenne, ja, ja. Dêrnei noch wol, ja, ja, dat wie sa, ja. Yn Ljouwert ja.
Ja. Dus foardat jo hjir nei ta ferhuze binne, ha jo earst noch yn Ljouwert wenne.
Ja, kloppet, ja. Dêromhinne wat, ja.
Ja, en ik ha even snel jo dossier derby hân en it gie op thús op in gegeven momint gewoan net mear goed. En toen ha jo en de bern hawwe derfoar keazen om hjir nei ta te ferhúzjen?
Uh, ja, ja. Ik hie it gas thús oanstean litten en dat kin natuerlik gebeure, mar ik wie it helemaal ferjitten en ja, toen ha de bern wol sein, no, dit kin sa net.

Twa moannen leau ik.
Twa moannen? Oké.

Ja, en no ja, ik ha even snel, jo sitte dêr op 'e linkerfleugel wenje jo no. Want jo ha bêst in grut appartemint hie ik sjoen.
Ja, it is reedlik, ja, ja.
Befalt it appartemint an sich wol in bytsje? Went it al wat?
Ja, ja, it is natuerlik net sa as thús, hè. Dat hast altyd, dat hast altyd, it útsjoch fan moai de greide.

Ja, nee, dit foldocht ek wol hear, dit foldocht ek wol.
Ah, dit foldocht ek wol, ja.

Ja, jo krije moarns ek help mei uh, mei oanklaaien ensa.
Ja, ja.
It brochje even.

Ja, it brochje is wol lekker.
Ja, ja. Mar goed, ik merk dat jo noch net echt hiele grutte sosjale aanloop hawwe.
Nee, nee. Ik sit foaral allinnich op myn keamer, ja. Ja, dat fyn ik toch wol lêstich. Ja, ik, ja, ik bin faker dingen kwyt en dan probearje ik dat toch even te ûnthâlden.

Dat wol toch net goed, dus dat, dêr bin ik de hiele dei wol mei beuzich.

Ja, kloppet, ja.
Ja, inderdaad.
Dus hè, ik merk dat jo, jo binne wat, no ja, jo komme it appartemint eigentlik net sa goed út want jo binne eigentlik bang dat jo gewoan dingen ferjitte.

Dan binne jo dêr wat eangstich oer.

Dat docht toch wat mei in minsk. Moarns mar de gerdinen iepen, mar jûns dan tinkst ja, bin ik der eigentlik wol út west? Dan fielst dy toch in bytsje swier en mar it is toch net sa as bûten.
Nee, nee.
Nee, nee.
Binne jo, hè, want ik wit oft jo, oft jo dat útlein is, mar op de grutte wenkeamer dêr, dêr ha se wol elke dei in kofjemomint.

En wêrom sa no en dan en net elke dei?

It is wol wer in soad.

No, nee, ja, tuerlik, it is hartstikke gesellich. Dêr net fan, mar ja, it is ek net dat ik sa'n leuk geselskap bin dêr.
Nee? Wêrom net?
No ja, ik fiel my dan sa swier en dan, ja, nee. Dat wol ik in oar, ja.
Dat wolle jo in oar net oandwaan.
Nee, ja, ja, it is dêr wol foar, mar ja, leaver, ja, nee. Ja, nee.
Mar jo sizze, ik bin net in leuk selskip, mar hat ien dat dan oait tsjin jo sein? Of?
Nee, dat nee, net letterlik. Mar dat, ja, dat krijst wol in bytsje mei natuerlik.

Ja, no ja, net fan hun, mar it is gewoan, do merkst it wol, do bist gewoan, ja, ach, ast dêr sitst en ja. Hoe moatst it sizze? De kofje smakke froeger toch altyd wol wer lekkerder, dus dan, as ik dat merk, dan ja, ja, ik tink, dat sjocht in oar ek wol, dat ik dat fyn.
Oh. Ja. Ja, jo ha ek net mear sa hiel folle, no, ik ha it idee dat jo it wol hiel gesellich fine, mar it is mear, ik ha.
It is ek gewoan folle, hear. It is in hiele soad, soad gesprekken en alles. Dat is wol folle, ja.

Mar jo fine it wol gesellich.
Ja, ja. Fyn it hiel noflik dat oaren even.

Meastal moat ik earst wol even bekomme. Ja, dan moat ik echt even bekomme, ja. Ja, ja. Duorret wol eventsjes, even in skoftke.

En hoe faak gean jo no presys nei it kofjemomint ta?
Uh, ja, no ja, om 'e dei miskien, in kear minder.
Oké, no, dat fyn ik noch steeds wol frij regelmatich as ik earlik bin.

No ja. No, ik ha, hè, ik hear jo oer bûten. Hè, se hawwe faaks ek wol dagbesteding dêr yn it gebou sels, dus dat se wat mear aktiviteiten dogge. Uh, mar ik wit ek wol dat der frijwilligers binne, dy't yn it fersoargingstehûs sels, dus dy't bijvoorbeeld inderdaad in blokje om gean mei jo.

Soene jo dat ek noflik fine?
Ja, dat soe wol noflik wêze. Ik meitsje graach even in kuierke, ja, ja. It ljocht even, deiljocht.
Ja, want hoe giet it rinnen?
No, it giet noch wol, mar ik merk wol as ik in blau plak ha bijvoorbeeld, dan bliuwt it wol, ja, myn wjerstân is ek net sa goed. Dus dat bliuwt noch wol faak dat ik my net sa lekker fiel, dat ik even, of even in ferkâldheid of wat dan ek. Ik kin der net goed oer, nee. It rinnen giet op sich noch wol goed, mar ik merk wol gau oan myn fuotten dat it wol, wol, ja, wol lêstich giet.

Oh ja, dat wie ek sa, ja.

Ja, dat wie dy term, ja.
Ja, litte we it dêr no mar net al te lang oer hawwe, want dat is natuerlik bêst wol fertrietlik dat jo dat hawwe. Hè, it hiele sykteverloop is ek fansels dat jo, hè, hoe langer oft de tiid trochgiet, hoe mear ferjitachtiger oft jo wurde.

Nee, ik wol sjen nei oplossingen. Mar bijvoorbeeld, hè, wat ik ek wol wer hear is de kofje smakket net sa lekker.
Nee, kloppet. Ja.

Nee, dat heart der dan ek by. De kofje smakket net sa lekker, mar de ierdappeltsjes en mei de sjú, dat is ek net mear wat it west hat.

In depresje. Hè, ja, in langere tiid fan hè, hiel neerslachtig wêze uh.
Neerslachtig.
Ja. Faaks is it noch wol wat in beladenere diagnoaze, mar ik wol it dêr ek wer net te lang oer hawwe, want dan sitte we hjir A noch hiel lang en B wurde je net better fan.

Mar it binne wol gelokkich dingen dêr't we wat oan dwaan kinne.

Hè, dêrom stjoer ik ek oan op it kofjedrinkmomint mar ek om even mei frijwilligers mei nei bûten ta te gean.
Oké. En helpt dat dan?
Sowieso helpt sinneljocht en bûtenljocht al hiel erch tsjin in mooglike depresje, mar it wekt ek dingen op sa as eetlust. Want ik sjoch ek yn 'e rapportaazjes dat jo tsjin de ferpleechkundige sizze, no, ik ha net sa'n honger.
Nee, nee. Ik ha inderdaad net sa'n honger nee. Nee, dat hiest al sjoen inderdaad, oké.
Ja, kloppet. En omdat jo op in dei net sa'n soad dogge, ja, krije jo ek gjin honger.

Mar as jo no even in blokje om gean, al is it yn 'e rolstoel, krije jo wol honger fan. Hè, dat, dat binne wol dingen dy't jo dêr wat mei helpe kinne.

No, fierders, ik hie it noch oer de buurthuiskamer. Dêr dogge se faak wat aktiviteiten.
Buurt, buurthuis.
Ja, dat sit dêr yn it gebou sels.
Oh, yn it gebou sels.

Dy seal, ja, ja. Ja, ja, glês, ja.
No, dat is de buurthuiskamer.

Dêr meie jo ek komme, omdat jo hjir wenje, meie jo dêr ek nei ta. Meie jo meidwaan oan 'e aktiviteiten.

En ik wit dat se yn, op 'e freed, yn it grand kafee op 'e benedenferdjipping, ha se in buorrel. Dus mei in advocaatsje en in bitterbal.
En wannear is dat?
Dat is op de freed.
Op de freed. Op de freed, oké. Ja.
Dat is ek wol hiel gesellich, toch?
Ja, dat is wol gesellich natuerlik. Ja.
Binne jo dêr alris west?
Uh, ja, ien kear, yn it begjin. Potsje kaarte. Ja, ja.
Mar toen tochten jo, no mar net wer? Of?
Ja, nee, ja, mar ik moast even bekomme natuerlik. En in hiele ferhuzing natuerlik, dus uh, ja, nee, it is, dêrnei is it der noch net fan kommen, nee.

Nee, nee.
It is ek wol allegear in hiel soad, hè?
Ja, ja.
giet der no gebeure, ja. Ja. Nee, dat snap ik. Mar soe it miskien helpe as ik, hè, yn dit, nei dit gesprek, even mei de liedingjouwende fan de ferpleging fan de fleugel dêr't je sitte, en even beprate fan no ja, menear soe it wol fijn fine, as der ris in blokje mei him om rûn wurdt? Hè?
Ja, dat kinst dwaan, mar wêr is dat dan foar?
It blokje om is even, hè, dan komme jo der even út.

Even wat sinneljocht.

En dan krije jo wer wat eetlust.
Dat is dan nedich, of?
No ja, hè, omdat jo sizze dat jo gjin eetlust mear hawwe en omdat jo, hè, toch wol, hè, wol wat neerslachtig binne. Bûtenlucht kin dan wol hiel erch helpe.
Oh ja. Neerslachtig, oh ja. Dat wie dat, ja presys, dan is dat dêrfoar nedich dan.
En, hè, miskien is it ek wol fijn, dêr sil ik even mei jo húsarts oer belje, miskien de ferpleechkundige dy't wat giet oer âlderen, hè, dêr yn 'e praktyk. Miskien ha jo dêr wolris mei se oer praat? De geriatrysk ferpleechkundige?
Dat komt my wol bekend foar, mar ik wit even net mear hoe't dat, oft dat sa hjitte, nee.
Nee, no, makket ek neat.

Want hè, dy is der ek folle mear spesjalisjearre yn dan as ik dat ben en dy kin jo ek faaks wat better en wat mear helpe mei hè, it neerslachtige.

en de mindere wjerstân ensa.
Nee, dat is ek wol sa ja. Ja, dat soe wol helpe
Ja, dat je even wat mear handvaten krije.
Dat ien even delkomt inderdaad.

Ja. Nee, dat is dan ek wol nedich. Nee, dat is dan ek wol nedich.
Ja, ja. No ja, en wat betreft dat mei it kofjedrinkmomint dêr yn 'e wenkeamer, dat soe ik gewoan moai folhâlde.
Ja. Ja, dat kofje, ja, ja. Dan wurdt it, ek al smakket it net? Priuwst it dan?
Ek al smakket it net.

Mar dan binne jo der toch even út.
Nee, dat is ek wol sa. Ja. Nee, goed.
En fierders, hè, hoe is it mei de bern?
Mei de bern, ja. Mei Jantsje en ja, hoe hjit, hoe hjit er no. Uh, Klaas? Klaas giet goed, Klaas giet goed. Jantsje dy, dy uh, ja, folgens my wol goed, ja.
Folgens my wol goed.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

Want ja, hè, jo sizze, of ik hie lêzen ergens, dat jo wolris mei de bern belje, mar sa faak kinne sy ek net delkomme.
Nee, nee, want se ha it drok. Nee, dat wie ek, nee, uh, se komme wol, mar dan net elke dei of net elke wike. Ik wit it net mear presys, mar yn ieder gefal, dat wie wol sa, ja. Ja, ja.
Ja, ja. Ja, no ja, hè, wat ik ek dwaan kin, is dat ik even in kear belje mei de bern. Hè, hoe't se, hoe't sy fine hoe't it mei jo giet. En even om te hearren oft se faak delkomme kinne of uh, hè, no, der binne ek allegear, ja, dit wurdt miskien wat in yngewikkeld ferhaal, mar ha jo wolris sa'n tablet sjoen? Sa'n lyts byldskermke?
Ja, sa'n skermke. Ja, ja. Op 'e, op 'e groep dan.
Ja, dy't jo dan op 'e skurte ha kinne, wêr't jo op tikke kinne?
Ja, dy is leau ik wol ergens op 'e groep of ergens, ja.
Ja, dy âlde froulju spylje der faak patience op.

Dêr kinne jo ek mei fideobelje.
Oh ja?

En dat, dat is dan in fideo'tsje dy'tst dan opnimst?
Ja, dan kinne jo, dan kinne de bern, kinne jo opbelje mei de tablet.
Oh sa, ja.
Hoege jo allinnich mar op it griene te drukken.

En dan sjogge jo de bern.

Op in byldskerm, ja. Ja.

Dêr kinne jo ek spultsjes op spylje. punten hân. Ik kin my wol foarstelle dat it jo wat oerrompelet. Sil ik oars even mei de, mei de ferpleechkundige dêr by jo op 'e fleugel even yn gesprek gean oer wat wy no besprutsen hawwe?
Ja, ja, dan is se even op 'e hichte.
En dat dy it even mei jo wer bepraat.
Ja, dat is goed. Ja, dan hoech ik fierder net

Oké, nee, nee, prima. Dan is it goed, ja, dan is it goed.

Ja, tankewol.
Geen probleem.